Ja, ik kom hjir foar de earen. Ik hear hast de hiele dei lûden. it bûnzet, it pipet, it fluitet bytiden en ik tink dat it kaam is mei âld en nij. Doe waard der by ús yn 'e strjitte in enoarm stik fjoerwurk ôfsketten, krekt doe't ik op 'e dyk wie. en ik wie der net op betocht. ongelooflijk, sa'n knal, de ruten rinkelen derfan. Ja, en eins is it nei dy tiid mis.
Oké, dus dan ha we it oer in maand as trije no.

Nee. Nee, ik ha wolris nei in konsert west en dan stie ik te ticht by de lûdsprekkers en dan, dan wie ik thús. No, dan pipe it noch in oerke, mar dan wie it faak ek wol wer dien.
Ik soe krekt sizze, dan jûns op bêd pipe it noch, mar dan de oare moarns, dan is it wol wer klear.

Ja. Mar dit bliuwt hingjen.

Nee. En sit it oan beide kanten? Of is it ien kant?
Nee, beide kanten.
Beide kanten.

Oh, ik ha noch net in gehoartest dien. Ja, dat wit ik earlik sein net.
Nee. De telefyzje hoecht net lûder?

En jo frou klaget net dat jo net lústerje?
Nee, ik leau it net.

Net oars as gewoan, dus.
Net oars as oars sis mar, nee.

Dus dat is fijn. En dat uh, piip, hearre jo dat no de hiele tiid of binne der ek, as jo drok binne, is it dan minder?
No, it is wol sa, as ik drok beuzich bin, dan, dan is it krekt of wurd ik even ôflaat, mar sadree't ik wer allinnich bin, of ik wol in stik skriuwe of ik wol lêze, ja, dan is it wer slimmer as earder.
En jo sizze, it pipet, it fluitet en it bûnzet.

Dat is nochal wat.
Ja. Ik ha it idee dat it wat ôfwikselet. Soms hear ik in fluit en soms tink ik dat ik de toanhichte hast bepale kin en ja, soms is it in piip, mar ja, ja, soms dan ja, is it yn golven in soart.

Echt in hiel lûde knal.

Ja. No, ik soe toch wol graach even yn dy earen sjen wolle.
Ja, is goed.
Dus, en dan meie jo rêstich sitten bliuwe, want oars dan moat ik in trepke ha om yn jo earen te sjen. Ja, no, as ik sa yn 'e earen sjoch, dan sjoch ik gjin ôfwikingen. Uh, want ik tocht, miskien is it trommelflues wol letterlik knapt, dat kin mei sa'n hurde knal, mar dat kin ik der net fan meitsje. Uh, der sit ek gjin prop yn, wat jammer is, want dat hiene we hiel maklik oplosse kind sis mar.

Dus dat is it net. Uh, en dan tink ik ja, sit it dan toch fierder yn it ear? Uh, roke jo?

Oh, gelokkich. Hoege jo dêr ek net mei op te hâlden. Dus uh, earsûzjen dat sa spesifyk nei in hurde knal ûntstiet, dan tink ik toch fan hé, wat is dêr. Uh, dat doar ik sa net te sizzen. Uh, en ik soe dêr toch wolris de KNO-arts om rie freegje wolle fan hé, kinne we hjir noch wat oan dwaan? Wy sjogge natuerlik in hiel protte minsken mei earsûzjen. Earsûzjen komt echt in hiel soad foar. Mar dan ûntstiet it faak geleidelijk en dan ha minsken of yn in fabryk wurke, of nei in hiel protte konserten west en dan ha se gehoorbeschadiging. Dat giet oer it algemien net wer oer en dêr moatte we mei leare leven. Uh, as it sa nei in hurde knal ûntstiet, dan soe it miskien noch in bytsje better wurde kinne, mar dat doar ik net te beloven. En dat, mei wat ik no sjoch, wit ik it ek net goed. Dus dêr soe ik de KNO-arts freegje wolle wat dy dêrfan fynt.

Uh, it neidiel is sis mar, we ha sokke lange wachtlisten, dus dêr sitte jo net moarn.
Nee.

Uh, no, dat. Ja, as ik dan op bêd gean, dan, dan, as it stil is, ha ik der it measte lêst fan. As ik op bêd bin, dan hear ik it. Dus ik ha it idee dat it, dat ik dêrtroch mar min yn sliep kom. Ik bin ek al op in leeftiid dat ik dan, no dan fal ik úteinlik yn sliep, mar dan moat ik der nachts wolris ôf, soms ek wol twa kear en ja, as ik echt brutsen nachten. En soms om ien of oare reden wol it noch wolris oerdeis dat ik even in knipperke dwaan kin.
Ja. Dus uh, we hearre dat fansels in protte. Minsken dy't sizze fan ja, ik kom sa muoilik yn sliep, want dan, as it stil is, ha ik it measte lêst derfan. Uh, it helpt om mei in uh, muzykje of wat dan ek, dan toch mar in radio by it bêd te setten. Uh, of in muzykje op 'e telefoan, makket net safolle út. Mar dat jo in oar gelûd ha, wêrtroch't dat earsûzjen nei de achtergrûn giet en jo wat makliker ynsliepe kinne.
Oké.
Uh, en, want dat is, it duorret noch wol trije, fjouwer maand foardat jo by dy KNO-arts sitte en it soe fijn wêze as jo dy tiid wat nofliker trochkomme kinne.

Dus in lûdsprekker neist bêd, Spotify oan en.
Ja, Spotify, of sis mar, sommige minsken dy fine it hearlik om yn sliep te fallen mei it gelûd fan reinwetter op in tinte.

Dus uh, as jo dêr sizze no, dat fyn ik in hiel noflik gelûd, dan kin ik my lekker nestelje en dêr wurd ik rêstich fan. It giet derom, jo moatte jo noflik fiele. Dus de lûden wêr't jo uh, jo noflik by fiele sis mar, dêr uh, dat opsette. No, en jo frou moat sich der ek wat noflik by fiele, as jo fan heavy metal hâlde en jo frou sliept dêr net op, dan ha we natuerlik, ha we dêr in probleem. Dus jo moatte it wol in bytsje op elkoar ôfstimme.

En it moat ek net sa lûd dat sy net sliepe kin fansels.

Want oars ha ik har oare wike op it sprekoere.
Ja, ja.
Dus dat moatte jo samen in bytsje sjen fan hé, wat fine wy in fijn, fijn gelûd uh, wat lûd genôch is om it sûzjen by jo te ûnderdrukken en net sa lûd dat jo frou net mear sliepe kin.
No, sy hat sels. Oh, telefoan. Sorry. By yoga-oefeningen, docht sy sels altyd fan dat whitenoise oan. Seelûden of de wyn troch de bosk, dat soart dingen.
En wat fine jo dêrfan?

Nee, mar sjoch, as dat gelûden binne wêrfan't jo tinke, dêr kinne wy noflik by yn sliep falle.
Ja, en ik fyn rein op 'e tinte ek wol fijn, ja. Dat idee. No, we besykje it in kear.
Ik soe krekt sizze, dat is dan, en dan moatte we ôfwachtsje fan wat seit de KNO-arts. Ik doar echt net te beloven dat dy it ferhelpe kin, mar omdat it sa spesifyk nei in hurde klap ûntstien is, ha ik noch in bytsje hoop dat der wat oan te dwaan is. Mar ik beloof neat.
Nee. No, dúdlik. Ik besykje dat, mei dat whitenoise. Jo wurde bedankt.